Sjoch, dan wurdt it in oar ferhaal. Mar it is foaral in kwestje fan útsiikje.
Oké, dus ik moat even. En hoe, ja, dat is natuerlik wol in fraach fan hoe lang stiet dêrfoar?
Ja, meastal giet de gryp nei in pear dagen, sakket it wat ôf. Sommige minsken ha toch wol wat langer lêst, foaral as it in hiele hevige gryp is, dan kinne minsken bijvoorbeeld in pear wiken noch in neisleep ha. Gean we net fanút yn jo gefal hear.
Nee, dat kin ik net brûke, dus.
Jo binne folgens my in hiele fitte man. Dus ik hoopje dat je der snel wer boppe-op komme. It is foaral rêstich oan, nim de tiid even en faak sakket binnen in dei of fiif wol wer ôf. Ja, en stel, jo wurde echt siker, jo krije it benaud, je begjinne folle mear te hoastjen, uh, je hoastje bloed op, bijvoorbeeld, of wat ik sei mei de kiel, je kinne, dat is altyd reden foar kontakt. En foar no is it in kwestje fan oansjen.
Oké, no ja, dat is al jammer, want ik hie eigentlik ferwachte dat ik eigentlik wat krije koe, sadat dat wat hurder klear wie, mar oké, dat is net oars.
Snap ik.

Ja, it kin gebeure. Ja. Dat ha je miskien mei de coronaperioade ek wol meimakke, ik wit net oft je dat hân ha?
Ja, dat ha ik fjouwer jier lyn hân, yn dy tiid, ja. Ja, dat hie ik trouwens net bot hân, want ik krige toen in melding op dy app, dat ik yn 'e buert west wie fan ien dy't it hie, en toen hie ik mar dy test dien en toen bliek út dy test dat ik it hie, mar ik hie dat oan mysels toen helemaal net fernaam.

Nee, nee, dy corona sels, dy, ja, dat is krekt, ja, ha ik dat wol hân? Mar dan ha ik dêr noait gjin klachten of symptoamen fan hân, no.
Dan ha je wol in goede weerstand, ha ik yn 'e gaten.
Dat hoopje ik, ja.
En ha jo de foarrige kear de grypspuit ek hân?

Nee. Want sis mar, dy grypspuit dan sjogge se faak nei de firussen dy't it measte foarkomme, dy't se ferwachtsje dat dy komme sille en ik hoopje dêrfan, hoopje wy natuerlik dat jo minder lêst derfan ha. Mar jo ha krekt in oar firus te pakken wierskynlik.
Wierskynlik al, ja. Dan hat it mei corona earst wol holpen en no mei gryp dus net.

Stel dat de koarts dus langer dan in wike oanhâldt of as je echt siker wurde, dat je gewoan echt je daaglikse net mear dwaan kinne, uh, ja, dan hearre we it graach fan jo. Mar ja, foar no, even yn 'e mand.

Oké, bedankt foar no.